No, goeiemoarn dokter. Ja, ik uh, ik bin hjir even, ik ha no al fiif dagen lêst fan hoastjen. En it hoastjen, dat giet mar troch en it wurdt hieltyd slimmer en ik, ik hoastje ek slym op. Ik fiel wat in drukkende en stekkende pine op, op it boarst. It boarst. ik fiel my benaud. Benammen as ik oan it hoastjen bin en it hoastjen, no, it nimt ek in soad enerzjy fiel ik. Uh, ik krij hieltyd wat mear lêst mei, mei it sykheljen. En no is it sa, ik ha, ik ha astma, dus ik bin wol in lyts bytsje bekend mei in benaud gefoel, mar it is toch oars as dat ik wend bin, dus ik tocht, ik moat mar even, ik moat der mar even mei hinne.

Ja, it sit benammen oan 'e rjochterkant.
Benammen oan 'e rjochterkant.
Ja, mar as ik hoastje, dan fiel ik it oer myn hiele boarst.
Oer de hiele boarst hinne, ja, oké. En sit it ek in bytsje mear nei boven of júst in bytsje mear nei ûnderen?
Ja, it sit wol, it sit wol wat heger.
It sit wat heger, en dan mear nei it midden ta of mear nei de uh.
No, it hiele stik eigentlik.
It hiele, hiele stik.

Dúdlik, dúdlik. Uh, jo seine ek fan no ja, al lêst fan astma. Uh, ha jo fierder noch longproblemen?
No, ik ha, ik ha wolris brongitis hân ek.

Uh, en, mar foar de rest net hiel bot. Ik moat wol sizze, ik rook wol, dat is net in goede gewoante, mar ja, ik rook wol. Mar dat ha ik de ôfrûne fiif dagen net dien, want it slagget net mei al dat hoastjen en de pine. Want dan nim ik ien hyske fan myn sjekje en dan hoastje ik de hiele brut derút, dus dêr bin ik no earst even mei kapt, mar ik rook wol.
Ja. Ja, goed om te witten, dat jo dêr ek earlik yn binne om dat hjir oan te jaan. Uh, en de slym, hoe, komt it der altyd by út en hoe sjocht it der dan út? Is it ek dik?
Ja, it sit wolris wat fêst, dus ik ha it idee dat it der kontinu sit en dat ik it kontinu ophoastje wol, mar it komt net altyd mei. It is wol in uh, ja, frij, frij tsjokke substânsje. Uh, it is wat, ja, klinkt wat smoarch miskien, mar wat grienich fan kleur.
Wat grienich, oké.

Goed om te witten. Uh, ha jo ek lêst fan in wat piipjende ademhaling noch? Of uh?

Oké. Goed om te witten. En as jo djip ynademje en wer útademje, docht it dan ek ekstra sear?
Ja, dat fernim ik wol.
En djip útademje ek?
Ja, beide kanten op, ja.
Ja, oké. Uh, oké. Uh, ferfelend. Uh, ha jo ek lêst fan, fan hertkloppingen?
No, net dat ik wit.

Uh ja, op bêd ek wol, nachts ek wol. Dan nim ik sa'n pufke dy't ik haw foar myn astma, mar uh, dat helpt net.
Nee, dan bliuwt de benaudheid.

Dan, ha jo ek net it idee dat jo dan yts mear adem noch krije, of?

Ja, wol twa kear nachts.
Twa kear, is dat mear as oars?

Nee, dêr ha ik gjin lêst fan.
Oké. En uh, no ja, jo seine al, benaud. Mar ha jo ek ynspanning dien de ôfrûne fiif dagen, of is dat überhaupt net?

Nee, net, it is him überhaupt net wurden, hè?
Nee, gewoan bin ik wol in sportyf man, mar no slagget it even net.
Ja, ek troch de benaudheid dan.

En uh, ha jo ek lêst fan dat jo, as jo rinne, dat uh, as jo in stikje rinne, dat jo lêst krije fan de benen, dat dat helemaal verzuurt?
Uh, no, mear fan algemiene wurgens sis mar. Dus de fuotten wurde wat swierder, mar it is sa dat dêr spesifyk de pine sit, mar ik fiel my gewoan hiel wurch.
Oké, ja. Ha jo ek lêst fan duzelichheid?

Ja, en dat giet fan momint op momint. Dus no even net, mar oer fiif minuten kin it oars wêze.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
Dan uh, gean ik no wol even lústerjen nei it, nei it boarst. Dus dan meie jo it shirt wol even útdwaan en dan, no, dan gean ik even, even lústerjen en dan lústerje ik, no ja, even nei de, nei de stikken, dus de twadde rjochts. En dan lústerje ik dêr even, no ja, hoe't, hoe't it hert klinkt. Dus de aorta, fanút de aortaboog lústerje ik nei it gerûs, dat klinkt allegear wol goed. Uh, ik lústerje om it hiele hert even hinne. Dat klinkt ek allegear wol goed. Uh, dêrnei gean ik even troch nei de longen. Uh, dus even rjochts bovenyn by de longen even lústerje. Uh, dat klinkt wol as yts mear gerûs dan uh normaal. En ûnderyn klinkt it hielendal folle gerûs. Uh, links hear ik it in stik minder. Uh, oké. Dan, ik ha no. Dan, ik ha no lústere nei de, nei it boarst. En uh, ik hear toch wol wat, wat gerûs oan 'e rjochterkant en dat klinkt wol echt hiel erch as in, as in longûntstekking. Uh, ja, dat is wol ferfelend foar jo tink ik, of net?
Ja, wat hâldt it presys yn, in longûntstekking?
Ja, ha jo dêr wolris fan heard? In longûntstekking?

No ja, in longûntstekking is eigentlik dat der, no ja, of in firus of in baktearje yn 'e longen sit. Uh, no bijvoorbeeld mei covid krije je ek, ha je in firus yn 'e, yn 'e longen sitten. No ja, ik kin sa net ien, twa, trije lústerje oft it in baktearje of in firus is wat jo no ha. Uh, mar ja, mei dat hiele grienige slym, tink ik wol oan in bakteriële ynfeksje. Uh, dus dat is.
Want as it in firus west wie, dan hie dus it slym in oare kleur hân?
Dan is it, dan sjocht it der faak krekt wat, dan is it faak wat, ytsje gieliger.

Dus uh, it is no wol echt, jo seine al, goed grien, dus dan tink ik oan in baktearje. Uh, dêrtsjin kinne wy antybioatika jaan, dus dan krije jo in kuer antybioatika mei. En uh, fierder dan dat, mochten jo de kommende dagen noch wol wer slimmer siik wurde en jo ha it idee dat it echt net mear giet, dan moatte jo sowieso even belje. Uh, dan komme wy noch even in kear del en dan lústerje wy noch in kear.
Mar hoe kin ik soks ynienen krije?

Ja, ik wurkje op in berne-opfang en der binne de lêste tiid wol in soad bern ferkâlden. Mar ja, bern binne eigentlik altyd wol, der binne altyd wol bern ferkâlden. Ik ha der eigentlik noait lêst fan hân, it slacht eins noait oer op my.
Nee, presys. No, it kin no wol wêze, dat it no wol op jo oerslein is en dat jo it wol opfong ha. Uh ja, dat is ek altyd in kâns dat it gebeurt. Uh, it hoecht net altyd sa te wêzen, dus mar ja, it is wol, it is wol sa dat jo oare minsken noch wol besmette kinne.
Ja. Ik tink altyd, ja, ik bin jong en sûn, dus it sil my wol oerslaan. Mar hat it my toch te pakken.
Ja, it is wol fijn dat jo noch jong en sûn binne, dat helpt wol in soad mei it herstel. Dus uh, jo sille wat sneller better wurde dan in âld, kreupel pake.
Ja en justerjûn wie it wol hiel slim, it hoastjen, en ik fielde my ek wat siik wurden en myn frou, dy hat juster uh, doe myn temperatuer even opmetten. En ja, ik hie wol in ferheging, ik siet op achtentritich sân juster.

Uh, dus ja, dat merk ik wol. En is dat, makket dat, jout dat in soad komplikaasjes der noch wer by? Of?
Ja, koarts is yn prinsipe goed foar jo. It momint dat jo in ûntstekking ha, sa'n baktearje kin dêr minder goed oer as de temperatuer wat heger is. Dus jo lichem probearret sels ek al de temperatuer wat omheech te bringen. Uh, dat is yn prinsipe goed, mar op it momint dat jo der wol lêst fan ha, dan moat it natuerlik wol wer wat nei beneden ta.
It kin net oprinnen bliuwe, toch?
Nee, as it te heech wurdt, dan wurdt it wol gefaarlik. Achtentritich sân is noch wol, is noch wol te dwaan. Uh, mar as jo der wol lêst fan krije, dan kinne jo in parasetamoltsje dertsjin nimme, dat uh, soarget derfoar dat de koarts wer wat ferleget.
En wannear sizze jo, as jo dat punt berikke fan koarts, dan moatte jo wer komme? Of nei it sikehûs?
Uh, as jo tinke fan no, it giet, it giet my no echt net goed mear en ik fiel my echt hiel belabberd en it ademheljen slagget my hast net mear, ja, dan moatte jo wol even belje. Tidens kantoaroeren gewoan nei ús ta, by de húsarts, en bûten de kantoaroeren kinne jo ek mei de dokterswacht kontakt opnimme.
Oké. Ja. Uh, en is it, soks, mei in longûntstekking, kin dat maklik weromkomme, of is it sa dat ast it ien kear hân hast, datst dan foarearst uh, no ja, resistint bist.
Uh, bist wol efkes resistint tsjin dat iene dat dy siik makket. Dus in hiel soad ferskillende firussen en baktearjen, dus dy iene dy'tst krekt hân hast, it ymmúnsysteem, dy wit dan fan hé, dit, dizze baktearje, dy heart hjir net, dus dy soarget derfoar dat it dan gelyk wer fuort is. Mar oare baktearjen en firussen, dat herkent dyn ymmúnsysteem noch net, dus dy moatte noch opnij ûntdekt wurde dat dat inderdaad in yndringer is yn de, no ja, bijvoorbeeld de long. Dus it kin wol wêze dat jo it wer ha kinne, dat kin absolút, dat kin wol binnen dizze tiid, mar.
Hoe lang kin it duorje foardat ik fan myn klachten ôf bin?
Uh, dat ferskilt echt hiel erch per persoan, hoe hurd it giet. It kin mei in pear dagen alwer oer wêze, it kin ek mei in goede wike, twa wiken pas ôfrûn wêze. Soms duorret it noch wol wat langer. Mar mocht it no oer dik trije wiken net, net oplost wêze, dan soe ik noch wol even wer weromkomme.
Oké. Goed. No, dan wit ik earst genôch. Dan moat ik no sa mar nei hûs en dan mar op bêd.

Goed. No, tankewol dokter, tige tank.
Gjin probleem.